Hoe slim is reuma?
No dat hinget fan derfan ôf hoe't je dermei omgean, hoe slim oft it is. Want it kin natuerlik wol wat organen oantaaste as je net sûn leve. Hè, je moatte wol sûn leve, je moatte wol nei in diëtiste om in goed fiedingspatroan te hawwen, en as je je dêroan hâlde, dan kinne je it keare. Kinne je it yn dy sin keare, je kinne it net keare, mar je kinne it wol keare om it minder te meitsjen. Hè, dat kinne je wol in hiel ein keare.
Ja, want kinne myn organen útfalle, of? 00:46 S: Nee, dat sil noait gebeure tink ik. Hè, ik bin gjin dokter, dus dat wit ik net, mar dat tink ik net. Mar ja, je binne beperkter. Dus je binne wat beperkter yn alles om te dwaan, dus dan kin it wêze dat je dan, sa't ik niis sei, dat je dan sels net echt de omdraaie kinne, fan ik moat bewege en ik moat sûn leve, dan kin it wêze dat je wol ergens wat mear lêst fan krije, dat kin. Ja, want kin ik ek op oare plakken as myn fuotten reuma krije?
Ja, dat kin yn 'e hannen ek komme, dat de fingers ek wat, uh, dat ringen net mear passe, hè, dat je kootjes wat dikker wurde, je skarnierkes. En fingers kinne ek wat bryk groeie, hè, dat kin ek hiel ferfelend wêze, want dan kinne je gjin potsjes mear iepen meitsje en dat sjogge wy ek wol, dat dat soms wolris ta problemen komt. Mar ja, dan kinne je wer helpmiddels brûke natuerlik. En mei it rinnen, as je âlder wurde, dan kinne je in rollator nimme of in stôk earst noch sa.
En wannear krij ik fergroeiïngen?
Dat witte je ek net. Dat hinget der ek fan ôf hoe't sich it ûntploait, de sykte.
En krij ik sowieso fergroeiïngen, of hoecht dat net per se?
Dat hoecht net per se, nee, nee, dat hoecht net per se.
En, uh, is it ek bekend wat de oarsaak is fan reuma?
De oarsaak is net hielendal bekend, nee, it is wol sa as jicht, hè, je ha dus ferskillende foarmen fan reuma, en ek jicht, dat hearre je dan ek wolris by âldere minsken, dy ha jicht. Dat is dan it ureum út de urine, dat yn it lichem achterbliuwt, dat soarget dan foar dy ontstekingen yn 'e gewrichtjes, faak yn 'e dikke tean of yn dat gewricht hjir by de foet, dat pynlik en read is. Is, en dat hjit dan jicht. en. En dêr is ek net hiel folle oan te dwaan. Hè, mar dêr moatte je ek ris foar nei in dokter.
Ja, en hoe kin it dan dat ik der lêst fan ha? Is dat gewoan tafal?
It is net erflik, mar it komt wol faker foar yn in famylje, mar se kinne de erflikheid net fine. Noch net.
En is der ek in medisyn foar?
Ja, dat sei ik, der binne medisinen lykas prednison en methotrexaat, dat wurdt foarskreaun troch in arts. Hè, as it noadich is, mar se besykje it natuerlik sa lang mooglik mei in ytpatroan, hè, en de leefwize te rekken.
Oké, want binne it swiere medisinen?
Dat binne frij swiere medisinen, ja. Hè, je kinne ek earst pynstillers brûke, hè, pynstillers, lykas parasetamol en ibuprofen en dat soart, mar as dat net mear helpt, ja, dan moat in dokter wat oars foarskriuwe.

Nee, nee, no dan is it inderdaad de tiid dat je nei in spesjalist gean.
Oké.